No, wolkom. Fijn dat jo der binne.

Uh, hoe is it?
Uh, no ja, ik kom hjir eigentlik omdat myn foet wat, wat dik wurdt sûnt juster en no, it fielt net sa lekker, dus ik tink, ik moat it toch mar even sjen litte. Ja, it is wat read en it wurdt wat dik en it kloppet en ik fiel my ek net helemaal lekker.

No, ik woe der dan eigentlik fuort wol even nei sjen.
Ja. No, ik hie wat in maklike broek oandien, ik tink, dan kin ik dy broekspipen sa omheech lûke.

Ja, oh ja. Ik sjoch it, ja. Fergeleken mei jo oare foet is dy wol dikker inderdaad. Ik fiel der even oan, hy fielt ek waarm.
Ja.

Oan in brutsen kût.
Ja, ja, wy hienen doarpsfeest en dat gie net helemaal goed. En úteinlik bliek der in breukje yn te sitten dus dat, no ja, dat moast dan operearre wurde. Ja.
En uh, dy operaasje allegear fierder goed gien?

Nee. Dus jo binne even net sa mobyl as oars, begryp ik.

Nee, ik sit wol wat in soad op it heden. Ja, dat moast ek, ik moast earst twa wiken rêst en dêrnei wer komme.

Ja, ik krige parasetamol mei yn ieder gefal foar de earste dagen, dêr moast ik it mei probearje. En uh, nee fierder net, leau ik.
Fierder net, oké.
Nee, nee.
En uh, ik seach ek yn de voorgeschiedenis dat je ek in kear earder, uh, in propke yn 'e foet hân hawwe?
Ja.
Twa jier lyn?
Ja, dat kloppet. Ja, no'tst it seist, dat is, ja, dat kloppet, ja.
En herkenne jo de klachten ek in bytsje dêrfan? Of is it helemaal oars?
Ja, it is wat nuver, omdat ik natuerlik ek in brutsen foet ha, dan is it wat nuver om, no'tst it seist, ja, ja, it liket, ja, miskien liket it der wol wat op.
Ja, oké. Hè, want omdat jo krekt operearre binne en mei wat ik sjoch, it is dikker, it is read, it fielt wat waarm, tink ik eigentlik wol in bytsje oan in propke yn it bloedfet. Hè, want jo binne wat minder mobyl west de ôfrûne tiid en in operaasje jout dêr sawiesa wat mear risiko op.
Oké.
Uh, is dat yts wêr ik oan tink, wat we dan dwaan kinne, is dat we mei in echo-apparaatsje uh, yn it sikehûs dogge se dat, dat se even sjen gean oft se dat ek sjen kinne yn de faten. Mar ik bin noch wol benijd, ha jo ek yts fan spuitsjes foar de bloedfertinning of tabletsjes meikrigen út it sikehûs?
Nee, dy ha ik yn it sikehûs wol hân, doe krige ik sa'n spuitsje inderdaad.

Elke jûn ientsje, mar dêrnei net mear.
Fan de suster krigen jo dat?

Oké, en dat ha se jo net meijûn?

Ha ik net meikrigen, nee.

Ja, nee, ha ik net meikrigen. Nee.

Nee, nee, dat ha ik net meikrigen. Oh, dat is wol stom. Ja, oké. En as ik dit no wer ha, bin ik dêr dan ekstra gefoelich foar ofsa?
Uh, dat wit ik eigentlik net. No, ik tink dat it op dit momint gewoan, uh, pech hawwe mei de situaasje, omdat jo krekt dy operaasje hân hawwe, dat is ekstra risiko derop. Je binne minder mobyl, dat is ekstra risiko derop. Dus yn 'e takomst, as jo goed folle bewege, net te lang stilsitte, foaral mei de fuotten goed bewege, dan soe ik sizze dat dat net per se ekstra risiko is.

Ja, ja. Ja, oké. Ja, want ferline kear moast ik ek sa'n, sa'n steunkous, sa'n strak ding om 'e foet ha. Moat dat dan no straks ek wer tinkst? Ja, we moatte earst miskien seker witte wat it is, mar uh.
Ja, dat kin wol inderdaad. Hè, as dy echt sa dik bliuwt, dan wolle se wol graach dat dat focht út uh, dat dat wer opnaam wurdt troch it lichem yn 'e bloedbaan en dan kin sa'n kous dêr wol mei helpe. Mar ik tink dat de earste stap bloedfertinners binne.

Oké. Dêr bin ik wol even mei beuzich dus, oké. Oké. En uh, no ja, dan moat dat mar. Ja. En fierder, kwa kontrôles, kwa bloeddruk ensa, dat is allegear goed, tinke je?
Uh, even neitinke, hear. Ja, ik mjit even de bloeddruk. Dy sjocht der goed út. Uh, ik sjoch yn jo dossier dat je stoppe binne mei roken, kloppet dat noch steeds?

Kloppet, ja.
Uh, en uh, ha jo ek noch de temperatuer mjitten fan 'e moarn tafallich?
Ja. Ja, nee, want ik wie net lekker, dus ik tink ik moat mar even kontrolearje hoe't it, hoe't it giet. En toen mette ik achtentritich ien. Dus dat wie krekt wat te heech tink ik. Net freeslik heech, mar, no ja.

Ja, dat, ja, en dat is wat lêstich natuerlik, want omdat it ek brutsen is, is it allegear wat gefoelich, mar as ik dan omheech kom, dan uh, en by it rinnen, dan docht it foaral sear. En as ik dan stilstean, dan falt it wol wer in bytsje mei.
Oké. Foaral tidens it rinnen is it echt pynlik.
Ja, ja.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
Ja, ja. Oké. No, dan moat it mar wêze. Kin ik my sa melde yn it sikehûs? Of moatte je in ferwiisbrief meitsje?
Ja, ik meitsje in ferwiisbrief tegearre mei de húsarts en dan soargje we dat jo, no, ik tink dat der fan 'e middei noch wol, dat it in goed idee is dat je fan 'e middei noch terjochte kinne.

No, ik stjoer no metien de brief, as jo even yn de wachtkeamer pleatsnimme, dan sil ik even belje, ek mei it sikehûs, en dan tink ik dat jo aanst wol dy kant op kinne. Ik sil even belje, en dan lit ik dat witte.
Ja. En mei ik sels wol autoride?
Uh, no, ik soe even freegje oft der ien mei kin. Miskien ek, hè, omdat it noflik is om yn it sikehûs ien derneist te hawwen as de dokter de útslach mei jo bepraat. Miskien moatte jo ek even bliuwe, dat doar ik net te sizzen, dat it wol fijn is dat der even ien by is.
Oké, no, dan sil ik drekst even hearre oft der iemand is dy't mei my mei wol.
Ja, yes.
Bêst. No, tankewol.
Oké.